Hartstikke nijsgjirrich, uh, no ja, hy hat gjin namme hè?

Jo soan komt hjir aanst by ús wenjen en no ja, foardat it safier is natuerlik, moatte we even witte fan no, wat is hy nedich fan ús? Uh, no, hoe wennet hy no? Uh, no, binne der dingen dêr't jim tsjinoan rinne? Uh, no, even sa, hè, koart even uh, no, en hoe binne jim derta kaam dat hy uh, by ús, no ja, moat komme te wenjen? Wie ik wol nijsgjirrich nei eigentlik.
Ja, no ja, sa'tst wol lêzen hast natuerlik yn it foarstikje, ja, ús soan dy is no njoggentjin en hy wennet noch altyd thús. Hy hat it syndroom fan Down, mar ja, we merke wol dat, ja, eigentlik, hy is der eigentlik wol oan ta om in stap fierder te dwaan en ik tink ek dat it hiel goed foar syn eigen ûntwikkeling is, dat hy uh, no ja, toch ek wat mear sjocht as allinnich hoe't it thús is. Boppedat, we wolle eigentlik ek net dat as wy aanst âld binne en hy soe altyd thúswenjen bliuwe, dan uh, ja, aanst dan komt der in kear in dei dat wy der miskien net mear binne en ja, dan is hy oer en dan moat er dan miskien noch ergens nei ta, en dat wolle wy seker net, want uh, dan is dy stap sa muoilik liket ús. Dus uh, we wolle eigentlik soargje dat er dêr toch wol oan went om uh, no ja, sa't eigentlik oare bern op syn leeftiid ek dogge, úteinlik, no ja, toch wat mear op himsels te gean, ja.
Want hat hy ek alris ergens oars in skoftsje al wenne? Of út fan hûs west? Of uh?
No, net echt wenne, mar hy hat wol, no, hy hat wol, sa no en dan hat er plakjes yn 'e wykeinen, dan giet er nei in soarchboerderij giet er dan ta en dan is hy dêr yn 'e wykeinen. En dan bleaun er earst, yn it begjin, wie er der allinnich oerdei, en letter bleaun er der ek wolris sliepen, no, dat kin dêr ek, dus dan wie der wolris in nachtje fan hûs. Dus uh, mar echt ergens oars wenje hat er noch net dien, nee. Dus dat is bêst in hiele stap, ja.
Ja, oké. Nee, want, hè, en as hy dêr út fan hûs wie en thús, no ja, docht hy, helpt hy in protte mei thús? Wat kin hy in protte sels? Kin hy himsels hiel bot rêde? Of uh?
Ja, no ja, it is natuerlik wol oars as in gewoan ien fan njoggentjin, mar hy rêdt him toch wol aardich. Hy uh, hy is in soad, no, wy wenje op in pleats, dus hy mei graach bûten wêze as er thús is. no, en dan is hy hiel graach gewoan wat oan it helpen op syn manier, dus uh, no ja, as we oan it meanen binne, dan is hy it wat oan it opharkjen en dat soart dingen. Dus dat docht er, dat fynt er wol hiel leuk om te dwaan, dus om bûten te wêzen. Wêzen, mar uh, ja, hy hat wol echt in hiel soad oanstjoering oerdei ek nedich, want ja, as we him moarns net út syn bêd weihelje, dan uh, ja, dan bliuwt er lizzen.
Oké, hy hat net in wekker en dan giet er beuzich?

Dat helpt niks, dan, nee, hy komt der net út, dus wy moatte him wol echt even op gong helpe moarns en we moatte him, hy kin him wol oanklaaie, mar, no, dan moat ik him wol eventsjes oanfiterje dat er dat wol docht. No, en klean sels útsykje ofsa, nee, it moat eigentlik wol foar him klearlein wurde, dan docht er it wol oan, mar it is net dat er sels yn 'e kast dat by elkoar siket. En dat is mei in hiel soad dingen gewoan, ja, de hiele basisdingen, hè, hy hat in hiel soad dingen toch wol eventsjes uh, nedich datst him deroan herinnerst dat er dat, dat er dat moat dwaan. En toskepoetse, no, even ûnder de dûs.

Ja en, uh, fynt er it maklik om help dêryn oan te nimmen? Of is dat mei jim makliker? Of hoe giet dat op 'e?
No ja, sjoch, dat is wol uh, no ja, thús is dat op sich, ja, it is in gewoante wurden, en uh, dus ja, dat is wol eins, dan sil it wol wenne wêze moatte, dat it ergens oars is. En ik merk wol dat er it ek by de soarchboederij, hie er dêr wol muoite mei. Dus as, ja, as it dan net echt tsjin him sein wurdt fan we gean dy helpen, dan uh, ja, dan giet er it sels net freegjen, nee.
Nee, dus dat binne wol dinkjes dy't we dan even mei him foarbereide moatte, uh, mar hy stiet dêr yn prinsipe net, it is net dat hy dan seit fan nee, mar ik kin it wol sels. Hy nimt it dan, as wy dan sizze fan no, hè, wy gean even uh, do giest dûse en we helpe dy eefkes, dan fynt er dat wol oké?
Ja, hy fynt it wol oké, mar it leafst net. Want it leafst wol er natuerlik it sels dwaan, dus hy kin ek wol dwers wêze dan, ja.
Want hoe is syn karakter even sis mar? Ast him sa omskriuwe, gewoan yn it kontakt uh, wat binne dingen dy't foar him belangryk binne yn it kontakt? Kinne wy gewoan, uh, no ja, sa dinkjes mei him beprate, of moatte dingen echt even foarbereid wurde?
No ja, dingen moatte wol foarbereid wurde. Uh, en hy is op sich wol reedlik iepen yn syn kontakten, dus dat is wol, wol fijn. Hy, hy hat ek bêst wol, hy kin wol aardich goed útlizze wat er wol en wat er net wol en uh, dus dat giet bêst wol knap.

Mar hy is ek wol hiel, hy kin ek hiel koppich wêze.

Dus uh, as er tinkt ja, hjir ha ik gjin sin yn, of dit gean ik net dwaan, dan, no, dan moatte je van goede huize komme om him dat wol dwaan te litten.
Dus uh, dat aktivearjende op sommige stikjes, ja, dingen dy't hy minder leuk fynt miskien.
Ja, dat ek, ja. Ja, dêr hat er helemaal gjin boadskip oan.

Ja. En uh, no ja, hy is dus oer it algemien bêst wol, hè, ast dingen dus goed mei him foarbereidst, is it bêst wol, kinst bêst wol hiel fier mei him komme en dingen mei him besprekke en útlizze sis mar. Uh, want begrypt hy alle, alle taal sis mar goed? Of hat hy, ja, wat is ûngefear, witte jim ek ûngefear wat syn sosjaalemosjonele?
Ja, no, sosjaalemosjoneel sit er tink ik op in jier of seis.
Oh ja.

No, it is toch noch bêst wol, ja, begrypt hy dochs bêst wol in hiel protte.
Ja, hy begrypt bêst wol, hy begrypt bêst wol wat, allinnich ja, hy reagearret gewoan sa no en dan hiel primêr dus noch. It is, ja, hy snapt it soms wol, mar ja, hy reagearret gewoan fanút syn alderearste gedachte, dat komt der.
Ja, dat is ek, as er dat net hie, dan sieten we hjir ek net natuerlik.
Nee, dat kloppet, dat past der ek wol hiel erch by, mar hy is wol, no ja, hy is wol yn dy sin, hy is bêst wol, no ja, hy hat bêst wol wat in wurdskat, dus op sich, dat is wol hiel fijn. Hy snapt ek echt, no ja, wol aardich uh, no, it is net dat allinnich mar dat er wurden brûkt of dat er se wit, mar hy, hy snapt it ek wol.

Dus uh, ja, it is wol, ja, it is wol, hy hat natuerlik wol syn beperkingen dêryn en inderdaad, en as er echt lilk wurdt, dan is it wol echt in jonkje fan seis sis mar.
Ja, is it dan echt wol stampfuotsje ensa? Of is hy?
Ja, dan giet it wol, kin it wol mâl gean soms.
Ja. En mâl gean, wat hâldt dat, sis mar, wêr moatte we dan oan tinke?
No ja, inderdaad, hy kin hiel boas wurde en as er echt hiel boas wurdt, dan is it ek wol, uh, no, hy rint ek hiel gau fuort. En dat is wol yts wêr't we dan wol rekkening mei hâlde moatte.
Want is hy dan, giet hy dan ek de dyk op ofsa? Of?
Ja, dan giet er fuort.

Dus as er tinkt fan no, uh.
Sûnder doel, gewoan fuort.
Gewoan fuort, ja.

No, dat is it alderbêste, want dan kinst him, it moaiste ast wat achter him oan komme kinst en him gewoan yn earste ynstânsje wol gean litst, mar datst him wol yn it sicht hâldst.

Datst witst wêr't er is. Dat is it alderbêste, want dan kin hy even syn lilkichheid kwyt en dan, want ja, hy rint fuort en foaral, no ja, hy wol eigentlik graach dat wy him wer fine dan úteinlik. Dus uh, dit hat er bêst wol in oantal kearen prestearre bijvoorbeeld, dus uh, hy hat altyd, no, sa'n horloazje wêrmei't er dan ús wol belje kin. Dêr sit sa'n, dus ja, dan bellet er ús op, mar ja, dat is, dat is natuerlik net de bedoeling. En ik wit ek net hoe't dat by jim wurket hear, mei sa'n horloazje, oft dat überhaupt mei en uh?

Uh, mar as hy bijvoorbeeld, want hy kin net mei in telefoan fideobelje?
Nee, dat fynt er te yngewikkeld. Mei it horloazje, dêr kinne, dêr sitte gewoan in pear knoppen op, en dan, no ja, hy wit gewoan, dat snapt er, fan no ja, dêr kin ik op drukke en dan wurde we belle, mar oars dan uh.
Ja, en dat, hè, mar dat is, uh, as it dan allinnich in mooglikheid is om ús sis mar te beljen, dan soe dat folgens my wol kinne, mar it is net, wy meie him net sûnder konsekwinsjes in horloazje omdwaan wêr't wy him ek op fine kinne sis mar.

Hè, net mei sokke GPS-funksjes, want dan, dan moatte we oare papieren ynfolje sis mar.

Mar dat moatte we even, dan moatte we even op maat de gesprekken fiere, omdat ja, omdat it ûnder de wet soarch en twang falt. We meie minsken net samar tracke en uh, omdat se by ús, ja, begeleid selsstannich wenje, uh, hè, dus ja, yn prinsipe, ja, as hy bekend is by ús yn 'e omgeving tot safier, moat hy him ek feilich kinne ferplaatse. Ja, en as hy dan lilk is, no sjoch, wy kinne wol, wy binne faak mei meardere minsken wol op lokaasje, dus no, mocht it foarkomme, dan tink ik dat ik ek wol yn 'e gelegenheid bin om achter him oan. Hè, mar as hy júst, as oars ús belje genôch is en hy kin fertelle wêr't hy is, dan.
No sjoch, hy bellet pas eigentlik op it momint dat er echt der sels, uh, no ja, oan ta is. Dus dat is bêst wol, dat kin hiel lang duorje, dus it is wol, ja, it moaiste inderdaad as je wol toch derachteroan gean, dat je him op in gegeven momint toch benaderje kinne. Mar uh, it is, ja, dan is hy gewoan even hiel boas. En op sich, hy wurdt net hiel fysyk.
Nee, hy begjint net te slaan of uh.

Hy sjocht ús net oan sis mar.
Nee, nee, of yn ieder gefal, hy hat it tot no ta noch net dien, dus ik hoopje dat dat no ek net gebeuren giet, mar dat fuortrinnen is wol in ding wat foar him, ja, wat bêst wol yngewikkeld is yn dy sin en dat docht er ek, no ja, hy hat it ek al in hiel skoft hast net mear dien, dus ik hoopje ek dat dat, ja, soms hoopje je dat se der wer wat oerhinne groeie, mar ja, dit is natuerlik ek wer foar him aanst in hiel oare situaasje. Dus it is.
Soms komme dingen dan wer werom, soms ynienen kin it ek wer hiel oars wurde, mar it is wol goed om te witten en, hè, want dan kinne we ús der wol even op foarbereide, dan witte we wol, wat kinne we in bytsje fan him ferwachtsje en ek, no ja, hoe moatte we dan ek even de jûn útsette sis mar, ik wol bêst deselde dingen dy't gewoan ek in mooglikheid binne om achter him oan te kinne rinne.

Uh, hè, dus degene dy't dêr de measte romte ta hat, dat dy dan nei him ta giet. En uh, mei it oangean fan kontakten ensa, hè, yn groep uh, mominten, hoe ferhâldt er him dêrta sis mar? Is hy, is it in sosjale jonge? Fynt er nije minsken ynteressant? Of hat er sayts fan oeh, no ja, dêr moat ik net safolle fan ha?
Uh, no, dat fynt er yn earste ynstânsje bêst wol lêstich.

Ja. Hy is wol sosjaal, mar hy hâldt net fan hiel grutte groepen, dus uh, dat is wol uh.

Uh, no, net iderien komt ek by de kofje hear, middeis út wurk wei, mar uh, soene we him dêrfoar motivearje kinne om oan te skowen, of hinget dat derfan ôf?
Ja, dat is miskien, ik tink wol dat er miskien even wat tiid ha moat.

Ja, of miskien inderdaad earst wat yn wat lytsere groepkes, dat er op in gegeven momint uh, toch wat, want tweintich minsken is foar him bêst in hiele grutte groep ynienen.
Ja. Se binne noait allegear tagelyk hear, want de iene dy hat sayts fan, hè, sommigen dy binne fjouwer oere al thús, sommigen fiif oere.

Sommigen dy hat sayts fan no, dy hiele ploech, dy kin my sketten wurde, ik drink in bakje kofje op myn eigen plak.

Mar uh, sjoch, hè, soms ha minksen krekt even in hantsje nedich sis mar, dat we him even útnoadigje fan hé, no, kom even gesellich derby.
Ja, no, dat kin wol helpe by him, want hy hat tink ik wol as er, no, hy sil net út himsels dêr sa hinne gean. Want hy hat tink ik wol as er, no, hy sil net út himsels dêr sa hinne gean, dat, dat, hy hat wol even suver even wat in hantsje nedich fan no ja, kom mar even mei en dan, no ja, as it earst wat gefaseerd kin, dat it net fuort yn in hiele grutte setting is mei in hiele grutte tafel mei in hiel soad minsken, mar dat it krekt wat lytser en wat beperkter, miskien mei in pear dy't wat tichter by him sitte dan. dan, no, dat soe him wol helpe kinne. want hy fynt it wol hiel leuk om kontakt te hawwen mei oaren en hy jout it ek wol oan dat er dat wol hiel graach wol, mar hy fynt it ek hiel yngewikkeld, want hy hat natuerlik foarhinne ek op skoalle, no ja, dat wie ek altyd bêst wol earst, hy hat earst op in gewoane basisskoalle sitten, no ja, yn 'e klasse wie dat ek altyd wol, ja, hy is toch oars as de oaren, dus ja, hy waard ek wolris pest, en der wiene wol oaren dy't dat júst wer net dienen, mar ja, der wiene altyd wol in oantal dy't dat wol ek dienen.
Ja. Je wolle it graach goed dwaan foar in oar.
Ja, en hy wol, mar hy fynt it, hy soe wol hiel graach freonen ha wolle. Dat seit er ek wol, ik soe wol hiel graach, no, en hy wit ek net sa goed hoe't er dat dan ha moat. Hoe't er dat dan uh.
En uh, want de freontsjes, hè, hy hat wol gewoan altyd wol freonen hân op skoalle?
Ja, no, hy hat in pear freonen yn 'e buorren. Mar ja, dat binne jonges dêr't hy mei opgroeid is en uh, ja, hiel earlik, dy jonges dy ha no natuerlik, ja, dy binne deselde leeftiid en no, se komme se noch wolris even by him en no, se nimme him wolris even ergens mei nei ta, mar it is, en dat is super, hartstikke moai, dat se dat, dat se dat dogge. Allinnich it is natuerlik uh, it is in oare freonskip foar hun ek as oars mei maten fan njoggentjin ûnder elkoar. Dus dat uh.
Ja, wis. Ja, mar hy wit wol sis mar hoe't er him hâlde en drage moat yn freonskip sis mar of yn kontakt mei jonges fan syn leeftiid?
Ja, no ja, ik tink dat it foar hun mear is dat se suver in soart jonger broerke hawwe dat se even meinimme as se ris even ergens in ritsje nei ta hawwe. Of se kinne op de trekker even ergens hinne, dan nimme se him even mei sa, mar it is, ja freonskip is.

Ja, it is natuerlik net in gelijkwaardige freonskip en ik tink dat hy dat hiel, no, dat soe er wol hiel graach wolle. En ek by ús yn 'e omjouwing, ja, hy hat it syndroom fan Down mar der sitte net, der wenje neist ús net minsken dy't ek bern hawwe dy't dat, dus ja, dat is uh.
Nee, dat is dan ynderdaad wol yngewikkeld.
Ja, no, en hy is dan wol op syn, no, op syn wurkplakje, mar ja, dêr binne ek minsken mei hiele oare problematyk, dus uh, dus dat is, ja.
Want watfoar wurkplak giet hy no nei ta?
Ja, hy sit op dit stuit, sit er ek by in buorkerij, is hy dan. Uh, no, dêr is hy wol oan it helpen. Dat is ek in soart soarchboerderij, dêr sitte ek bern mei hiele oare, mei autisme, uh, problematyk, dus der sitte, dat groepke is hiel divers. Der binne, dus ja, dêr hat er dan, kwa leeftiid soe it wol reedlik passe moatte, mar kwa, ja.
Helpfraach sis mar.
Ja, is it hiel ferskillend. Dus echt hiel erch oansluting hat er net by dêr.
Want soene jim dêr dan ek nei sjen wolle? Nei in wurkplak? Hè, oft dat passend is? Of? Want sjoch, dêr kinne we natuerlik wol by helpe, want we ha hjir dan wol in pear, no, selde hearen, dy binne wol in bytsje âlder, mar dy ha foar deselde, ja, want op in gegeven momint, hè, ik hear jo oer bern, it is natuerlik no aanst wol in man. It klinkt wat raar, want hy is noch mar njoggentjin, mar uh, ja, hy wurdt ek âlder en hy giet no aanst natuerlik op himsels en uh, ja, wy sizze, wy ha it ek altyd oer wurk. Hè, do giest oan it wurk, do dochst dagbesteding, fyn ik altyd in bytsje.

Hè, mar dan soe it wol moai wêze as it wol ek in plak is, ja, dat toch ek dan noch oanslút op, ja, op miskien wat mear gelijkgestemden. Wat mear jonges, selde ynteresses, leeftiid.

Ja, jim sille natuerlik foar in hiel grut iepen, hè, dus it is ek in protte.
wêr soe er goed passe, dus dat is inderdaad, no, dat is de earste, dat wie de earste hobbel al. En no ja mar ja, inderdaad, it is miskien wolris goed om dêr toch ek nochris in kear, ja, hy giet gewoan, hy is net.
Hy hat der sels net safolle lêst fan.

Uh, hè, we ha no wol in aardich byld fan him, en uh, no, even sjen fan hoe is dyn dei, wat hast inderdaad, no, konkreet nedich? Uh, no, hoe ûntwikkelt dat sich ek fanút thús nei hjir? Uh, en as er gewoan wend is oan it hiele spul en hy hat syn draai wat fûn, dat we dan nochris in kear sjogge nei wurk. As dat dan inderdaad noch steeds uh, itselde sa is.
Ja, nee, miskien is dat inderdaad, ja, dat moat er sels ek wolle op in gegeven momint. Dus ja, do hast gelyk, miskien is dat ek wolris goed, om dêr ris even, no, nochris even mei in frisse blik nei te sjen.
Of as er wol ris even mei dy jonges praat, hè, dy't dêr dus ek foar in soortgelijke keuze stien ha.

Dus dat kinne we altyd noch, dan litte we dy earst gewoan even iepen, want oars helje je miskien ek alle fêstichheid wol by him wei, dat is ek wol in bytsje sneu. Dat moat ek net.

Ja, fynt er it spannend?
Hy fynt it hiel spannend en hy, ja, hy fynt it ek wol muoilik, oan de iene kant fynt er it ek wol hiel stoer en oan de oare kant fynt er it ek wol hiel, no ja, hy hat wol graach, no, hy wol hiel graach dingen sels en selsstannich wêze, want hy sjocht dat ek om him hinne, dat oaren dat dogge. En uh, mar ja, oan de oare kant, fynt er it ek gewoan hiel lêstich en.
En dat is it ek gewoan.
Ja, en hy kin syn eigen beperkingen dêryn soms ek net hiel goed ynskatte, dus uh.
Nee, en dat sil de tiid dan ek leare moatte, hè, en ja, wy sette earst gewoan safolle mooglik yn op, no, hoe't jimme it no thús dan dogge. Hè, wat ik no heard ha en ik tink dat it dan ek in bytsje de tiid it fierder leare moat. Hè, wat ja, miskien uh, moat er wol wat mear ûndersteuning by it húshâlden ha bijvoorbeeld, mar lukt it him úteinlik mei de tiid wol om sels fan bêd te kommen. Je witte net wat it sich bringt, hè.

Ja, dus ik tink dat dat ek noch in bytsje de ûntdekkingsfaze wurdt. En ik tink dat natuerlik ek it spannende, ja, wa trefst dêr aanst, no ja, no hat er natuerlik alle dagen gewoan heit en mem, en uh, dêr by ús is it iene deis my, de oare kear is it myn kollega en no, moarns en middeis is iemand oars. Uh, en oerdei binne se natuerlik dan noch oan it wurk. Dus, uh.

Uh, no ja, no is it moai waar, dus dan binne der noch wolris guon, dy sitte even yn 'e tún, en hè, want we ha ek wol in pear bewenners, no, dy roke dan natuerlik en ja, soms noadiget dat út om wat by mekoar te klieken en soms ek net. Uh, no ja, dus as hy dêr, as er it leuk fynt, dan kin hy faak, no ja, dat fynt elkoar wol wat.

Kin hy dêr wol by oanslute en soms dan wolle we inderdaad wolris even mei sa'n ploechje even te jeu-de-boulen. hè, want dat is wolris wat wikseljend. De iene kear is it hiel gesellich, no, soms hast ek wol in pear opruiers dertusken en dan wurdt it ek wolris in bytsje, no ja, ús tsjin de begelieding. No binne we wol wat wend, dus op sich, makket net safolle út, mar uh, no, dus dan probearje we se wol wat, no ja, ôf te lieden en even echt in posityf momint derfan te meitsjen dus no ja, dan giet even ien even echt wat mei hun ûndernimme. No, we ha wolris even, we ha eigentlik alle jûnen wol even in groepke dy't te kuierjen gean. Gean, uh, dêrneist gewoan ek de yndividuele lieding noch, hè. jûns even ek dat rêstmomintsje. Uh, no, hun searje sjen, sjoch. Sjoch, as hy gewoan jûns ek in fêst patroan hat, wêr't hy it gewoan hiel goed op docht en no, as wy dêr net te folle yn ûnderbrekke moatte en dat is foar him goed, dan is dat ek sa, hè. wer nedich. Dus, want sommigen, dy treffe we om njoggen oere even foar even skeare en toskepoetse. Sommigen sit ik om njoggen alwer noch even te praten, hoe wie dyn dei, no, hast wat dingen dêr'tst tsjinoan rinst? Hoe is it fierders? Dus it is echt hiel bot ôfhinklik fan syn behoefte.

En hoe giet it aanst as er by jim wennet dan? No, want jim, no ja, hy is natuerlik njoggentjin dus uh, yn dy sin is hy ek al, no ja, grut, allinnich, no, wannear binne der oerlismominten, eventueel ek noch mei ús? Of hoe giet soks?
No, we ha ien kear yn it jier, sis ik altyd, it grutte soarchplangesprek, mar yn prinsipe binne we eigentlik it hiele jier wol mei dy trijehoek beuzich sis mar. Hè, as der dingen binne, as jim dat ek fijn fine natuerlik, dan, dan, dêr kinne we ek ôfspraken oer meitsje fan wat fine jim fijn? Wolle jim dat we gewoan regelmatig even belje hoe't it giet? Of wannear oft jim tsjin dingen oan rinne of wy? Dat we dan even kontakt ha. Uh, hè, want foar in hiel protte bewenners is dy trijehoek gewoan enoarm belangryk, dus uh, ja, as we dan, mar dat fynt syn wei tink ik ek wol even, dat is ek ôfhinklik fan iedere behoefte, mar ast it hast oer, no ja, echt de offisjele gesprekken sis mar, dan is it dus ien kear yn it healjier even in evaluaasje en ien kear echt in grut, no ja, dat iderien der by is, hè, ús ortopedagooch, de manager ensa, om echt it soarchplan te besprekken. En uh, yn 'e tuskentiid, dan ha we noch wolris koart in, ja, wat in lytser overlegje ek mei de ortopedagooch. Mochten we yn 'e tuskentiid ergens tsjinoan rinne, hè, dan binne der lytsere cliëntenoverleggen en as it nedich is, dan noadigje we de âlders of oare betrokkenen dêr ek wol by út. Mar uh, ja, it is ek dus ôfhinklik fan hoe't it sich ûntwikkelt. no, wêr leit jim behoefte, wêr leit it, wat ha wy fan jim nedich, of jim fan ús, hè. En om dat sa goed mooglik fuort te setten sis mar. Dus uh.

Nee, no, ik bin hiel benijd.

Hoe't it, hoe't it mei gean sil. Ik fyn it ek wol, it liket my in hiel raar idee as it aanst, ja, je ha sa lang yntinsyf, no ja, op him past en dan, ja, giet dat aanst, ja.
Ja, mar it is wol, jim kinne altyd delkomme natuerlik, hè, it is net dat hy uh.
Nee, nee, seker net, it is net dat er
Nee, dêrom. En uh, hè, as hy wykeins, as jim sizze fan no, hy mei ek noch wolris even in wykein útfanhûs komme en al dat soart dingen, dat moat ek altyd trochgean en ik bedoel, jim moatte ek net om ús bepaalde dingen ôfsizze. Nee, hy hat ek gjin eintiid dat er thúskomme moat nei in feestje of weet ik veel wat.
Oh, dat hat er ek net iens. Nee.
Nee, want it is syn hûs.

Hè, en as hy it fijn fynt om bijvoorbeeld even in berichtje te dwaan nei de begeliedster, ik bin der wer, hè, dan is dat goed, mar uh.
Mar dat hoecht ek net, nee, nee.

Ja, hy komt toch ek by de ruten del sis mar, as hy thúskomt, dus dan ja.

Jawol.
Nee, no ja, dat binne inderdaad, dus ja, we sille sjen hoe't it allegear, hoe't it giet en uh.
Ja, bin wol benijd hoe't it aanst losrinne sil, hè.
Ja.

Ik soe sizze, as it appartemint klear is, dan moat er mar gau nei ús komme.